Goeiemiddei.
Goeiemiddei.
No, jo sjogge der net lekker út.

Ik fiel my net lekker. Ik ha al trije dagen koarts en ja, ik fiel my sa slûch en ik ha safolle lêst fan pineholle de hiele tiid. Uh, ja, en ik ha dus ek myn temperatuer gewoan metten en dat wie wol achtentritich en in heal. Achtentritich punt seis, sels. En ja, dêrneist ek noch spierpine en in hiel soad hoastje, dus it giet net sa lekker mei my.
Nee, nee.

Hè. Eigentlik hiene jo moai yn bêd lizze moatten, hè.
Ja, dat hie ik wol wollen, ja.
Ja. Ja.

Hè, want ja, eins klinkt it wol wat as in gryp, hè, dat hearsket op dit stuit ek wol.

Ja. Jo fiele jo echt siik, hè?

Ja. Echt. Myn bern wiene ek al siik in wike lyn. Uh, ik tink dat se my miskien ek wol oanstutsen ha.

Ach, ja. Ja. No ja, dat soe natuerlik hiel goed kinne, hè, dat dat uh, dat jo it fan jo bern ek krigen ha.

En as ik it goed begryp, hè, dan ha jo koarts. Achtentritich fiif, pineholle, uh, spierpine. Uh, jo hoastje ek.

Hè, noch oare dingen wêr't jo lêst fan ha?
Nee, dat is it eins wol. Dat ja, it is bêst in soad eins, bêst in soad klachten, mar.
It is ek wol genôch, hè, mar. Wêr't ik wol benijd nei bin, is binne jo ek benaud of?
Ja, wol in bytsje. Soms wol in bytsje, ja. Ja. Ja, de earste dei noch net, mar ja, dat ûntstiet stadichoan de hiele tiid mear natuerlik. Ja.

No, eins gewoan in hiel soad rêst pakke. Uh, ik brûk sels gjin medisinen mar ja, natuerlik rêst pakke en alles wat natuerlik goed is, sa as efkes wat tee drinke en gewoan betiid op bêd en goed ite. Uh, mar ja, dêrneist niks kwa medisinen of sokssawat.

Hè, om jo wat minder ferfelend te fielen. Hè, want dat helpt tsjin de pine en it helpt faak ek om de koarts wat te drukken, dan fiele jo je wat minder siik. Hè, en yn 'e regel, ik wit net oft jo noch tocht hienen oan yts fan antybioatika?
No, ja. Eins wol. Ik, ja, ik wol witte oft ik antybioatika ha mei en welke en hoefolle? Ik sit der wol oer yn natuerlik.

No, we sille sa earst even it ûndersyk dwaan. Hè, mar yn 'e regel is it sa dat by echte gryp, hè, dan helpe antybioatika net, omdat it toch in firus is, hè, dy't alle klachten feroarsaket.

En antybioatika, dy helpe eins allinnich mar foar baktearjen.

Dus dy dogge niks op firussen. Dus ja, it spyt my yn jo gefal, mar dêr ha jo op dit stuit, hè, net safolle oan.

Eigentlik komt it derop del dat jo foaral útsiikje moatte.

Ja. Mar soe ik noch trochferwiisd wurde meie nei in bloedûndersyk? Want ik ha wol lêzen dat dat wol kinne soe, mar kin dat? Mei dat?

Hè, want op basis fan wat jo no oan ferskynsels ha, kinne we eins wol de konklúzje lûke, hè, dat jo de gryp ha. En as we op dit stuit bloedûndersyk dogge, no, dan sjogge je faak wol wat ôfwikingen, hè, fan ontstekingsferskynsels of hè, in bytsje bloedearmoede. Mar dat heart eins by it siik wêzen. Hè, dus it makket net dat we dan ek oare dingen dogge as dat we no dwaan soenen.

Hè, as it sa is dat jo langer siik bliuwe, jo knappe net op, hè, nei twa, trije wike binne jo eigentlik noch net wer hielendal yn oarder.

Hè, dan moatte jo eins altyd even wer komme. Hè, want dan kin it wêze dat der miskien dochs noch wat oars oan 'e hân is.

En dan kin it wol wichtich wêze om even wat fierder ûndersyk te dwaan, hè.

Ja, uh, in gryp, hè, meastal duorret dat dan sa'n fiif, seis dagen dat jo jo echt min fiele, hè, en dan kinne je dus inderdaad wat jo dus ek sizze better even jo rêst pakke.

En dêrnei kin it ek wol wêze dat jo noch in skoftke wat wurch binne.

Hè, dat jo noch net wer helemaal de âlde binne. Mar dat is dan wol uh, gewoan. Hè, dan kinne jo wol sjen fan hè, hoe fiel ik my. Hè, kin ik wer oan it wurk? Of, ik wit net, watfoar wurk dogge jo?
Uh, ja, fan alles.

Ik freelance, dus ik doch echt fan alles, ja.
Ja. No ja, mar dan moatte jo even foar josels sjen, hè, as jo je alwer wat better fiele, hè, dat jo tinke dat jo wol funksjonearje kinne. Hè, en as dat net slagget, no ja, dan moatte jo noch wat langer útsiikje, want dat is eigentlik, hè, wat der gebeure moat. Even goed útsiikje, hè.
Oké. Ja. No, dan sil ik dat dwaan moatte.
Ja, no. In protte betterskip, hè.
Ja, dankewol.